Sportyf derhinne fytse en dan.
It is ek in bytsje dûbeld, hè, om mei in auto nei in sport te gean, dan tinkst ja goh. Ik kin ek in blokje om gean, op de fyts. Uh, nee, dat snap ik wol.
Soe dat troch dy covid komme kinne, dat it dan hingjen bliuwt?
Ja, dat kin seker. Dus we moatte sametien mar ris even sjen. Wat, wat hoopst dat ik gean dwaan?

Nee. No, it is sis mar, we kinne fansels bloedprikke. Uh, en dan kinne we sjen nei oarsaken fan vermoeidheid en dan sjogge we altyd even nei bloedearmoede, in oantal oare dingen dy't der meispylje kinne. Uh, mar ik kin net in longcovid bijvoorbeeld, kinne we net yn it bloed fine.

Dus dat kin net, en.
En in foto fan 'e longen ofsa? Falt dêr wat te sjen?
Dus dy gean we seker meitsjen, oer it algemien sjochst dêr kwa longcovid net safolle op. Mar no hast ek astma, dus ik tink dat it goed is om in foto te meitsjen. Uh, ien belangrike fraach hie ik noch net steld. Rookst?
Uh, nee.
Gelokkich. It skeelt, dan hoechst der ek net mei op te hâlden. Dus, uh, meastentiids by in longcovid, sjogge we neat op in foto, en dan ha minsken toch klachten, mar op in foto sjogge je dan neat. Uh, dus ik woe eigentlik toch even nei dyn longen lústerje en dan meist dyn bovenlichem wol even bleatmeitsje en dan gean ik even lústerjen. No, uh, ik ha even lústere nei de longen en dy klinke prachtich. Dus it pipet net, it kreaket net, dus dêr kin ik op dit stuit net safolle fan meitsje. Dat past ek echt by de longcovid. En by astma ha we ek, as minsken echt yn in akute astma-oanfal sitte, dan hear ik wolris wat, mar tuskentroch hearst eigentlik noait ôfwikingen oan de longen, dus. Ik tink dat it hiel goed is dat we sizze fan no, we gean even in foto meitsjen, we gean bloedprikken. En datst dêrnei wer weromkomst en dat we dan sjogge fan komt der wat út? No, dan moatte we dêr wat mei. Komt der neat út, dan moatte we der ek wat mei fansels, want dy foto en dat bloedprikken sille dyn klachten net fuortgean litte, dus.

No, wat belangryk is, is datst sis mar goed dyn rêst nimst. Dus op tiid nei bêd, goed ite, sûn ite, goed drinke, goed drinke, hiel belangryk sis mar. Uh.
En gjin buorreltsje bedoele jo? Dan bedoele jo.
Do meist echt wol sis mar sa no en dan.

In buorreltsje drinke mar kofje, tee, wetter is fansels folle better. Uh, ik soe net elk wykein in krat bier drinke, dat, dat is net hiel ferstannich sis mar.

Mar ast seist fan ik gean in kear lekker iten en ik wol dêr in wyntsje by drinke, of ik ha in feestje en ik wol in pear bierkes ha, mar doch it gewoan net te mâl.

Mar dat, dat mei prima. Mar probearje sa sûn mooglik te leven en nim echt dyn rêst yn, yn acht. Uh, en dan nei ôfrin fan de foto gean we sjen, uh, want ik tink datst der miskien in oar pufke by ha kinst. Uh, en uh, no, dan moatte we sjen, der is in longcovidpolie, oft we dy dêr ek nei ta ferwize moatte om in programma te meitsjen, om dy wer op 'e rit te krijen. Want faak is it hiel yngewikkeld om dat sels wer op te bouwen sis mar. Dat moat namelijk echt wol ûnder begeleiding. Do moatst, wy wolle faak te gau, dus dan dogge we te folle en dan binne we wer sa wurch, dat we eigentlik wer twa stappen werom.

En dan bist dêr vervolgens wer bang om it wer opnij te besykjen, omdat it de foarrige kear sa tsjinfoel. En mei profesjonele begeleiding, dan sjochst datst dat hiel rêstich opbouwe kinst en dan, ja, we moatte toch sjen sis mar, krije we dy oait wer op it âlde nivo, dat doar ik net te beloven.

Mar kin it, kin it better?
Hoe lang kin dat proses dan duorje? Hoe? Wannear soe ik wer oan it wurk kinne?
Dat doar ik net te sizzen. Uh, dat, sjoch, we gean earst bloedprikke, foto's. No, oer in wike ha we dy útslaggen wol sis mar, dus dan kinne we dêr dan fierder it plan meitsje. Uh, mar dan, ast sa'n trajekt yn giest. No, dat duorret, bist namelijk net de iennige, dus we ha wachtlisten.
Nee, dat wol ik wol leauwe, ja.
Dus we binne earst afhankelijk fan dy wachtlisten en dan, ast it programma startst, ja, it is net sa dat ast ienkear by in fysio west bist, datst metien wer drave kinst sis mar.

Dus uh, ja, trije, trije, tot.
Ja, in bytsje rêstich baantsjes lûke, dat soe wol moai wêze.
Trije tot seis maand sis mar.

Soe ik wol gau rekkenje vrees ik.
No ja, it is net oars. Binne der ek medisinen foar ofsa spesifyk foar dit? Of is dat?
Nee, it is sis mar, as dyn longen toch heftich reagearje, dan ha we wol soms pufkes wêr't minsken it goed op dogge, dus ekstra pufkes neist it.
Oh, oare pufkes hiest, hè?
Oare pufkes, ja. Neist de salbutamol. Uh, mar fierder ha we dêr hielendal gjin medisinen foar.
Dat is jammer, hè. Moatte se dat noch ûndersykje?

Sille we it sa earst dwaan?